Hoi, goeiemoarn. Ja, ik bin hjir omdat, ja, ik ha astma mar ik merk dat ik de lêste, ja, eigentlik twa jier, dat it wat slimmer wurden is. Uh, dat ik echt lêst ha fan ja, ademje, sykhelje, uh. Uh, en it jout my foaral echt in benaud gefoel. Uh, ja, en ik hear soms ek in bytsje in piipjen. Piipjen, ja, as ik ademje. dus dat is ek goed om te sizzen, tink ik. Ik ha ek jûns dat ik faak hoastje moat, dus dan wurd ik wekker en dan ja, dus it hat tink ik effekt op myn sliep, op myn ritme.
Dat snap ik, ja.
Ja, uh. Ja, even sjen. Neffens my ha ik, ja, it wurdt foaral slimmer ûnder ynspanning, dus mei sport, as ik te kuierjen gean. En dan ynienen is it ek foaral dat ik ek hoastje mei slym. En dat hie ik earder net echt sa faak. Uh, ja. Dus it fielt wol asof it ympakt hat op myn deistich libben, dat ik net sa faak mear sporte kin of dat ik wat mear rêstich oan dwaan moat en dat, ja, fielt ek net sa noflik eigentlik. Dus fandêr bin ik hjir hjoed.
Ja. En do bist dus eigentlik al bekend mei astma, dat is al in kear fêststeld wurden? Troch middel fan in longfunksjetest?

Oké, dan sil ik even it dossier derby pakke.

Ja. En ik sjoch, do brûkst op dit momint gjin pufkes, hè? Foar de astma.
Uh, nee.
Nee. Mar yn it ferleden wol brûkt, hiest dêr toen ek baat by?
Uh, ik tink it wol, ja. Ja.

No, ik tink foaral, twa jier lyn is wannear't it slimmer wurden is dan earder. Uh, mar foaral echt de lêste moanne. Of sis mar, ja, de lêste twa jier ha ik wol it gefoel hân dat ik minder dwaan kin of dat it gewoan wat irritanter wurdt, mar ja, foaral de lêste moanne dat it echt, ha ik echt in gruttere ympakt sjoen, en foaral ek dat it wat oars is. Dat ik slym sjoch as ik hoastje.
En hast ek koarts hân? Of bist griperich west?
Uh, ja. Ja, de lêste moanne wol foaral, uh, en ik ha ek, miskien is it ek handich om te sizzen dat ik ek heakoarts ha. Tink ik.
Oké. Ja, want ik sjoch, brûkst wol noasspray foar de heakoarts, mar we namen gjin pufkes. No, it liket my goed dat we even de longen belústerje. Ek omdatst seist fan no ja, ik ha natuerlik koarts hân, bin wol griperich west, hè. Moatte we even útslute dat it net in longontsteking ek is. Je meie wol even by my komme, dan sil ik even hearre.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
Dan sil ik even, meist wol even djip sykhelje. It is wol even in bytsje kâld oan 'e foarkant, mar no, dan sil ik de achterkant noch even belústerje. No it heart fierders inderdaad wol skjin, dus ik fyn gjin tekenen fan in longontsteking. Uh, ik hear wol wat, ja, wat crepiteren oer de longen sa't we dat neame, hè, dus dat it wol, de astma is wol wat aktueel op dit momint. Uh, wat my sawiesa ferstannich liket is dat we dy in luchtwegverwijderaar jouwe, dus in pufke. Datst yn ieder gefal dat brûke kinst op it momint datst seist fan ik gean sporten, datst it sporten ek úthâlde kinst, datst dêr, hè, dat we as it ware de luchtwegen wat rommer meitsje, datst wat mear lucht hast om te sporten. Uh, mar omdat it no toch wol op en del giet, is it miskien toch wol handich om der ek standert in pufke by te dwaan. Mar eigentlik wol ik dan earst noch even wer in longfunksjetest dwaan, om te sjen fan no ja, foardat we dêrmei starte, foardat we dêrmei starte, wat is it bêste om mei te starten? En dat kin hjir gewoan op 'e praktyk. Ik kin je dan eventueel ek foar ketensoarch oanmelde, ja, dat seit jo miskien niks, mar dat is puer fan, ús praktykûndersteuners dy wurde betelle út ketenzorg en as ik jo dêrfoar oanmeld, dan krije je it ek gewoan fergoede fanút, hè, dan kostet it gjin eigen risiko, want dan falt it ûnder dat programma. En as ik jo trochstjoer, of as ik de longfunksjetest sa doch, dan giet it fan jo eigen risiko ôf.

Ja, dan jou ik je yn ieder gefal noch even in fragelist mei, dat je dat fan te foarren noch even ynfolje kinne. It is miskien ek handich om noch even te sjen op thuisarts.nl fan hè, ja, herken ik dizze punten ek allegear? Uh, dat kortdurend pufke jou ik jo yn ieder gefal even mei, dy meie je ek gewoan tot fjouwer kear deis, meie je dy wol brûke. Mar we starte dus dy langwerkende even op it momint wannear't we dy útslaggen ha fan de longfunksjetest. Dan witte we even, ja, witte we even wat mear welke, kinne we wat gerichter de medisinen jaan. En dan beynfloedet dat ek net de longfunksjetest.
Oké. Klinkt goed. En dan fjouwer kear per dei moat ik dan?
No, it is eigentlik allinnich wannear't je it nedich ha, wannear't je sizze fan ik bin benaud, hè, as je bijvoorbeeld moarns út bêd wei komme en je tinke oeh, ja, ik ha der in hiel protte lêst fan of mei de heakoarts, hè, dat wol natuerlik ek wol, nim dan even in pufke. Mar dan wol tot maksimaal fjouwer kear deis. Hè, of as je sizze fan ik gean te sporten, of ja, mei de heakoarts, ik gean even bûten beuzich, dat je dat fan te foarren even nimme. Dat kin dan al in hiel soad skele.

Ja. Klinkt goed, ja.
No, dogge we dat.